No, goeiemiddei. Ja. Ik bin hjir, want ik bin knap siik. Ik ha de test dien fan koroana en ja hear, posityf. Dus.
Hienen jo noch in test thús te lizzen?

Okee. En sinds wannear spilet dit sa?
Ja, sjoch, ik krige, ja, in dei as trije lyn dat ik tocht fan no, slûch, min, stiif, ja. Hiel, foaral, gjin enerzjy. Dat wie eigentlik de aldergrutste klacht.

En mei ik freegje wêrom't jo no test hawwe? Want je hoege no natuerlik net mear te testen.
No ja, fjouwer jier lyn ha ik it hân, en toen bin ik der ek bêst siik fan west, en ek al hie ik toen wol faksinaasjes hân, sa siik as in hûn, en ik tink fan ja, wat ik no ha dat liket derop, dus no ja, ik hie noch sa'n test lizzen dus ik tink, ja, dan sil it toch wol koroana wêze en gjin gryp.

Uh, no ja sa't ik sis foaral in ferskriklik gebrek oan enerzjy. Ja, en eigentlik dat is it foarnaamst. Gewoan sa min pudding.
Ja. Jo kinne niks. No klinke je ek wol reedlik benaud as ik je sa praten hear. Je kinne eigentlik net folledige sinnen prate, kloppet dat?

Ja, ja. Dat wie trouwens fjouwer jier lyn folle slimmer hear, mar no ek wol wer wat. Ja.
En je binne dus eigentlik hiel bang dat it wer sa heftich wurdt as fjouwer jier lyn.
Ja. Mar toen, dat moat ik wol sizze, toen wie it wol in ferskil, want toen begûn it hiel heftich en no begûn it wat foarsichtich wurdt it eigentlik iderkear wer slechter.
It nimt steeds wat ta. Want as ik jo sa hear, jo kinne eigentlik net folledige sinnen prate. Kloppet it, kinne jo noch wol by de trep op komme? Of nei de wc ta, of is dat hiel swier?

Jo hawwe it goed te pakken ha ik yn 'e gaten. Ja. En foaral kribelhoast, of echt mear in fêstsittende hoast, wat je sa benaud makket?
It is in kribelhoast. It is echt dat je iderkear wer hoastje moatte, krekt oft, losse je der ek neat mei op. Ja.
En ek tot oerjaan ta, want sommige minsken moatte der sels fan spuie?
Nee, dêr ha ik no net safolle lêst fan, nee. It is echt dy allemachtige wurgens.
Okee. En wat is de fraach eigentlik dy't we no.
No ja, binne dy faksinaasjes, binne dy der no noch? Of hie dat moatten? Of wat is eigentlik de stân fan saken mei dy koroana no?
Ja, snap ik. Tafallich ha ik fan 'e wike heard dat de faksinaasjes noch steeds dien wurde. Yn oktober leau ik wer, mar dêr hawwe we no natuerlik niks oan.
Dêr hawwe we no neat oan, nee.
En mooglik dat je him dan net iens hoege, want je bouwe no al ymmúnstoffen der tsjinop. Jo binne wol benaud, mar it is foaral kribelhoast dat jo, dêrtroch hear ik no net direkt alarmsymptomen gelokkich. En eigentlik binne alle regels oer corona binne ferfallen. Dus jo meie gewoan út hûs at je je der goed by fiele, at dat lukt.

Nee, dat kin ik my foarstelle. It fielt ek wol hiel dûbeld, dat fyn ik sels ek altyd. In oantal, pear jier lyn mocht ik net iens nei bûten ta en no mei opiens alles mei gewoan wer ek al hawwe je it. De measte minsken teste ek net iens, dus, ja it is in ôfwaging fan wat fine je der sels fijn yn.
Ja, no ja. Goed, it sil oerbetterje moatte, ik wit it oars ek net. Want ja, der is dus neat foar eigentlik.
Nee, corona is in firus der is toen jierren lyn ek al mei, mei alle sikehûsopnames, der wie toen ek net in middel wêr't dus echt geweldich fan opknapten. Dus it is foaral yts wat tiid noadich hat. Ja en stel, it nimt dus hielendal ta, of je binne sa benaud dat je gewoan net mear de trep op komme kinne, of je hoastje bloed op, je wurde allinnich mar siker dat is altyd reden foar kontakt.

Ja, ik ha gjin sin oan iten, it smakket nergens nei, ik rûk ek neat, dus nee, it is echt weardeleas.
No ja, wol belangryk om lytse bytsjes te bliuwe iten. Soms priuwt it iene nei niks, mar sommige oare dingen kinne je miskien noch wol in bytsje priuwe. Wol belangryk om wol lytse bytsjes te bliuwe iten want it lichem moat natuerlik ek net hiel bot ferswakje.
Nee, nee, nee, dat probearje ik wol, mar it is hast tsjin it sin omdat ik inderdaad gjin smaak ha.

Ja, dat doch ik wol, ik soargje der wol foar dat ik in soad wetter nim, ja, ja.
Ja. Want jo pisje noch wol in pear kear per dei?
Ja, ja, dat noch wol ja.
It is net hiel donker fan kleur.
Nee, dat is gewoan normaal fan kleur.
Dat is even belangryk om te witten want je kinne ek útdrûge reitsje natuerlik. Want jo hawwe ek perindopril sjoch ik, dat is in fochtôfdriuwer, dus ja, it is wol belangryk om dêr bewust fan te wêzen. It ferleget jo bloeddruk ek wêrtroch't je wierskynlik wat sneller dûzelich binne neffens oars.

En mei paracetamol falt it wol reedlik te ûnderdrukken?
Ja, ja. Seker. Ja.
En foaral útsiikje.
No, it is net oars. Ja.
Ja, ik ha helaas net de oplossing.
Nee, jammer dat der neat tsjin is, nee.

En mocht it, hearre we dat fan jo.
No dat dogge we, ja.
Kinne we hjir earst mei út de fuotten?

No, tankewol. En ja, ik hoopje fan net oant sjen, dêr komt it eigentlik in bytsje op del.
Nee, kloppet, leaver net inderdaad mar is it wol noadich dan te finen.
Ja, seker dat. Seker dat. Ja, dat dogge we.
Is helemaal goed.